Sa stiif, as je dan wekker wurde?

Oh ja. En as je dan even oan 'e gong binne?
No ja, ja, giet wol yts better as moarns, mar docht noch altyd wol, is altyd wol pynlik. Ja.
En ha jo der ek wat foar brûkt? Dat je sizze fan oh, ik ha pynstillers hân, of wit ik folle wat.

Dogge je der ek yts mei, mei dy pine?
Ja. Folgens mij, nee, ja, ik probearje foaral in protte te beweegjen. Húshâlden te dwaan ensa, yn 'e tún in bytsje beuzich.

Helpt wol in bytsje, mar uh, ja, ik wol foaral witte, ja, moat ik my no ek soargen meitsje? Want, ja, ik hear, ik fiel wol om my hinne dat bêst wol in protte minsken, dy krije lêst fan reuma. No, as ik dan dy klachten hear, dan tink ik no, miskien is dat foar my ek wol sa.
Ja. En ik sjoch dat de knokkels ek al in bytsje feroare binne.

Binne jo ek koartsich ofsa? En binne jo ek wurch?

Ja, dat is wier.
Ja, ja, ja.
En uh, en dy skulfers. Wêr sieten dy sa hinne?

Dus ja, op allegear ferskate plakken.

Ja, ja. Hiel, hiel bot.
Ja. Uh, ja witte je, jo seinen fan oh, miskien, aanst is it reuma, want dat sjoch ik om my hinne. En, ja, sjoch, ik bin gjin dokter natuerlik, dus ik bin ferpleechkundige, mar dan soene je even nei de dokter ta moatte om te hearren fan oft it reuma is. Reuma is wol in, it is wol in, der binne echt hiel folle ferskillende foarmen fan reuma.

Mar wêr komt dat troch dan? Dy reuma?
Ja, dat witte, binne se noch net, sommige, omdat se sa ferfoarme binne, witte se net presys, elke foarm is dan wer oars natuerlik.

Mar reuma is wol in, uh, is yn sommige gefallen in auto-ymmúnsykte. En in auto-ymmúnsykte is dat it lichem tsjin sichsels, tsjin syn eigen lichem fecht sis mar.

Dat klinkt net bêst.
Nee, dat is, nee, dat uh. Mar dêr kinne je wol, en dêr heart dy, dy jokteplakken dy't je ha by de earmtakken en achter by de holle en uh, by de nagels, hè, dy binne wat ferfoarme en ferkleure, binne wat giel. Dat kin der ek wol wat by hearre.

It kin by in bepaalde type reuma hearre.

Soms is reuma, kin ek wol erflik wêze.

Of ein fyftich.
Mar dat soene je, witte je, as je dan, stel je voor, je gean nei de húsarts, en de húsarts dy stjoert je dan troch nei de, dy kin jo trochstjoere nei de reumatolooch of nei de ynternist, en dy kinne dan bloedprikke om te sjen oft yts erflik is.

Ja, want stel, it is wol reuma, wat uh, wat krij ik dan? Want ik wol eigentlik net nei in fersoargingstehûs ofsa.
Nee, nee, dat snap ik.
Dat liket my mar neat. Ik soe graach.

Ja, jo wolle selsstannich bliuwe. En witte jo, it belangrykste is natuerlik dat jo goed, goed ite en jo seinen, ik bin yn 'e tún oan it wurk. In bytsje goed bewege is altyd belangryk. Dus dan is it ek, ek al binne dy gewrichten, dy binne pynlik en dy binne miskien read en wat, op in gegeven momint kinne dy gewrichten ek fergroeie. Dus dat kin ek sear dwaan. Dus bewege is altyd hartstikke goed.

Altyd bewege.
Ja, want dat, as dat net mear kin, dan ja, it klinkt in bytsje krú, mar dan hoecht it, dan hoecht it net mear.
Nee, hè?

Want jo seinen, in ferpleechhûs, dêr wol ik eigentlik net hinne.
Nee, absolút net.

Mar ja, safier is it ek noch net hear.

Ja. Want ik, ik krij no wol in bytsje help yn 'e hûs natuerlik, mar ja, ja, goed, as it kin, wol ik graach alles sels dwaan.
Ja, ja. En watfoar help yn 'e hûs krije jo?
Ja, in bytsje uh.

Ja, in bytsje mei it skjinmeitsjen sa no en dan. Mar goed, it is natuerlik ek sa it kin, goedkeape help. Dus Ja, mar kin it ek minder wurde? Of wurdst?

It kin wol minder wurde.
Dus net allinnich mar foarútgong.
Witst, it is wol dy reuma yn 'e hannen, of yn 'e knibbels, of yn 'e gewrichten, wêr't it ek is, dat kin natuerlik minder wurde. En jo seinen sakrekt fan goh, wat kin ik dertsjin dwaan? No ja, uh, we seinen krekt al fan hè, jo kinne nei de húsarts gean.

Dat kinne pillen wêze, it kinne ynjeksjes wêze, it kin salve wêze foar dy skulfers op 'e, op it fel. Hè, dat kinne, dat kinne jo salve foar krije. Dus der binne ferskillende manieren om dy reuma tsjin te gean. En in uh, en in halt ta te roppen, dat it stoppet, of dat it wat fertrage wurdt.
Oké. Mar it kin fertrage, mar kin it ek wer omdraaid wurde?
Nee, je genêze der net fan. Je genêze net fan reuma. Dus it bliuwt altyd by jo.
Ja. Oké. En jo seinen krekt dat uh, it noch bêst wol lang duorje kin foardat ik nei in fersoargingstehûs gean moat hjirfoar, mar wannear, wannear soe dat punt der wêze?
As je nei in, no witte jo, as jo nei in fersoargingshûs ta geane, dan moatte jo hast ynfalide wêze.

Want minsken, dy wurde net sa snel mear opnaam yn it fersoargingstehûs.

Dus froeger wie it wol folle makliker, mar tsjintwurdich, dan moatte jo nei de gemeente ta om in uh, of moatte jo nei it CIZ ta, om in WLZ oan te freegjen. Ik wit net oft jo dêr noch ynformaasje oer ha wolle, oer WLZ.

No, dat is Wet Langdurige Zorg yn it Nederlânsk. En dat is de, dan wurdt der sjoen fan hé, wa binne jo en watfoar soarch ha jo nedich.

En dan wurdt der, sjoch, jo kinne no noch wol rinne, en jo binne op 'e fyts en jo binne yn 'e tún oan it wurk. Mar stel je voor dat je net mear rinne kinne, je kinne net mear allinnich op de wc, of jo ha help nedich by it iten, of jo sitte as in snikker yn 'e rolstoel, mar dat sit mei de reuma, sit dat net sa hiel, dan giet it net sa hiele snel hear. Dan ha jo kâns dat jo yn in ferpleechhûs opnaam wurde kinne.

Mar ja, witte jo, jo seinen sels al, dat wol ik eigentlik net. Dus jo kinne gewoan hiel lang thúsbliuwe.

Wenjen bliuwe, mei de help fan 'e thússoarch.
Ja, oké. Ja, want dat, no ja, sa lang't ik mar wat selsstannich dwaan kin, fyn ik it noch wol bêst. Wat kin de thússoarch foar my, foar my betsjutte yn dizze, dit proses?
No, stel je voor, jo ha, no binne jo noch reedlik goed, of no giet it goed, en stel je voor, jo moatte ynjeksjes ha, foar de reuma of foar de psoriasis, dan kin de thússoarch jo helpe om, de thússoarch kin jo dy ynjeksjes jaan. Dan hoege jo net spesjaal nei de húsarts te.
Wat is dat, psoriasis?
Psoriasis, dat is ek wer in auto-ymmúnsykte. En dat is, dan krijst uh, dat hat ek uh, wer yn kontakt is it mei de reuma. Mar dat is ek, dan hat dyn fel, dyn hûd, dyn fel, dyn hûd, dy, uh, dy produsearret sneller sellen, hûdsellen.

Dus dan stjert, hiel folle hûdsellen stjerre ôf sis mar.
Soe dat ek mei dy skulfers wêze kinne dan?
No, dat. Wat seist?

Dat binne dy skulfers, ja. By de earmtakken.

Ja. Dat jokket ferskriklik. Ja, dat is echt hiel, hiel aaklik. Sommige minsken ha it yn 'e earen. En sommige minsken ha it yn 'e wenkbrauwen. Mar ja, achter op 'e rêch ha minsken wol plakken en yn it hier.

Dus it is echt hiel aaklik. Aaklige psoriasis. Mar we hiene it krekt oer de thússoarch, hè, mar de thússoarch kin ek by jo, by jo komme as jo bijvoorbeeld help nedich ha mei it waskjen.
Mei dy ynjeksje, oh ja, ja.
En gewoan mei dy ynjeksjes. Mar jo sizze fan ja, as we sa'n, ik ha muoite mei it dûsen, omdat ik dy kraan net mear omdraaie kin fan 'e dûs en dan kin de thússoarch jo helpe mei it dûsen.
Mar kin ik dan net gewoan oanpassingen yn myn hûs meitsje litte? Gewoan maklik, krekt as by in ynfalidetoilet.

Dat kin ik toch sels dwaan.
Dan kin in ergoterapeut, ja mar, soest de ergoterapeut, soe ek by noch by je kinne.

Want bijvoorbeeld mei in boesgroentsje, asto reuma hast, dan kinst dyn fingers, dy kinne hiel muoilik bewege.

Júst. Mei in boesgroentsje mei knoopkes, dan kin sa'n ergoterapeut, dy hat faak hiele leuke helpmiddelen om dyn boesgroentsje.
Ah, dus it is der wol, oké. Dat is wol, dat is wol moai.

Dat je thús wenje kinne. Of dat it wol folle aangenamer, folle handiger, ja, dat it gewoan lekkerder is om thús te wenjen.

Presys. En, en hoe kom ik mei dy ergoterapeut yn kontakt? Of ja, ik fyn it allegear lêstich, myn dochter wennet yn it bûtenlân dus dy kin ek net altyd helpe. Hoe giet dat dan yn syn wurk?
No, dat kinne jo gewoan yn 'e, folgens my yn 'e soarch uh, by de syktekostefersekering, ha jo altyd trije kear dat de ergoterapeut gratis by jo komme kin.
Oké. Ja.
Dus dat is eigentlik ideaal. Dus sa'n ien kinne jo gewoan belje fan no, kinne jo ris even by my komme. Fan dit is, dat is myn probleem. En stel je voor dat jo mei it rinnen of mei it sitten, dat se sa'n trippelstoel, hè, stel je voor dat it rinnen wat muoiliker giet, kinne se jo helpe mei om in goede rollator út te sykjen of in stoel, in trippelstoel sa't we dat neame.

Dan kinne jo sitten bliuwe en dan kinne jo wol rinne. Kinne jo wol wat fan de, fan de keuken nei de keamer fuortbewege.
Ja, ik tink dat dat noch net nedich is, mar ja.

Dus dan, dan is soms in podolooch ofsa, hè, dy kin sjen fan hé, watfoar skuon ha jo, en oft jo oanpaste skuon ha of kinne jo ek gewoan, hè, yn hoefier ha jo oanpassingen nedich yn 'e skuon.

Ja, ja. Oké.

Ja, ja, nee, dat is wier. Moatst altyd mobyl bliuwe.

Ja. Uh, ik ha noch wol, dit hat al wol bêst wol holpen, mar ik ha noch wol in oare fraach, want ik ha ek bêst wol folle lêst fan pinebúk. Hat dat der ek mei te meitsjen? Of is dat eigentlik in hiel los yts?
Pinebúk. Jo ha pine yn it liif, seinen je?
Ja, mar ek yn 'e búk.

En wêr yn 'e?
Ja, dat sit in bytsje yn 'e midden. Oan de sydkanten soms.
Oh. En as jo derop drukke, of gewoan de hiele dei? Of as jo lizze, of as jo iten hân ha?
No, it is foaral, nee, it is de hiele dei, mar it is wol, as ik derop druk, dan docht it wol, fielt it wol ekstra pynlik.

Dat is wol regelmatich.
Ja, mar it is foaral, ja, ja, mar it is wol, it stekt wol altyd. Ja, of hat it dan niks mei dy reuma út te stean?

No, moat ik mar ris nei de húsarts.
Even sjen hear. Uh. Ja, de reumatolooch hiene we it al oer hân en de dermatolooch, hè.

De podolooch. De ergoterapeut.
Ergoterapeut.
De fysioterapeut.

Ja, dat is soms ek noch wol.
En wat kin dy dan foar my betsjutte?
No, miskien eventueel wat oefeningen dy't jo, sadat jo wat liniger bliuwe. Of dat jo dy, wat jo, hoe't jo no binne, dat jo net fierder achterútgean.
Ik moat toch gjin yoga dwaan ofsa?
Nee mar, nee? Net ris probearje, yoga?

Moaie muzyk derby.
Nee, nee.

Sweverich gedoch.
Ja, hè? Nee, dat is niks foar jo. En uh, oh ja, we hiene it ek oer de nagels, hè.

En uh, ha jo kalknagels? Of dat net?
Ja, se binne bêst wol brokkelich en giel.

Dus ja, dat klinkt wol as kalknagels.

Wat dan?

Mar ja, dat is natuerlik foar dy nagels ek net sa lekker. En foaral as jo kalknagels ha, dan giet it, ja, dat docht wol sear natuerlik.

Ik ha lêsten ris in kear in tip heard fan ien, fan ast kalknagels hast, doch der nagellak oerhinne.
Nagellak.

As man zijnde, as ienentachtichjierrige man, moatte jo even nei de Kruidvat foar in potsje nagellak.
Mar dat kin ik toch net, kin ik toch net opdwaan? Ik kom amper by de skuon.

En foar de knibbels en miskien kinne jo de foet wol op 'e sitting fan 'e stoel krije.
Ja, presys.
Sa, dat is allegear wol linichheid.
Ja. Nagellak, nagellak, ja. Moat net gekker wurde.

Wetter en jittik.

Tsjin de kalknagels.
No, ik ha wol heard fan bakingsoda, dat dat it in bytsje losweaket, mar jittik?

Ja, ja. Oké, no, ik sil der ris nei sjen.
No, mar yn alle gefallen, mar dy kalknagels, is wol hiel aaklik. Ja. Dat is niks oan.

Ja, ja. No, jo brûkten fierder gjin parasetamol of oare pilleboel, hè? Foar de, foar de pine.
Nee.
Nee, hè?

Nee. En as jo, kinne jo, as jo te rinnen gean, dat kinne jo noch sûnder rollator ensa? Jo ha gjin rollator?
Ja, ja. En ik gean ek noch bêst wol faak deropút mei de, mei de fyts.
Oh ja.
Dus ik probearje wol te bewegen.
En hoe is jo, ha jo ek kontakt mei de buren ensa? Hoe is, stel je voor dat jo help nedich ha.

No, dan is it altyd handich as jo wat kontakt mei de buren ha of mei de minsken op 'e buert.
Ja. Ja, nee, ja goed, ik probearje it wol in bytsje. Want uh, no, myn dochter ek, dy wennet yn it bûtenlân, ik ha net noch famylje yn 'e buert dy't helpe kin. Dus uh, ergens miskien wol.
En sitte jo op uh, op kaarten ofsa?
Kaarten? Nee, ja, oh, sa.
Dat je op sa'n manier kennissen ha.
Ja, ja. Miskien in bytsje klaverjasse ofsa.
Oh ja. Mar de, want jo seinen fan oh, thússoarch, no, ik tink op dit momint, kin de thússoarch net safolle foar jo dwaan. Hè, ik tink dat der no, dat jo it bêste uh, hè, mei de klachten dy't jo ha, fan dy skulfers op 'e earmtakken en by de earen. En de pine yn 'e earms en de knokkels, bewege docht sear. Soms is it ek fijn om moarns yn 'e, hè, dingen binne stiif en krebintich miskien as jo, as jo oerein komme. Dat jo dan moarns in waarme dûs nimme.

Ik ha ek wolris heard dat minsken in sauna oanskaften as se dan reuma hienen. Dat wie dan wer spierreuma. Dat se dan de sauna oanskaften, sadat se yn 'e sauna koenen. Dat de spieren, hè, dit is dan, der binne ferskillende soarten reuma, mar foar de spierreuma, dat se dan yn 'e sauna sitte.
Oké.
Dat it de spieren lekker soepel hâldt.
Oké. Hat dat dan ek sin as ik lêst ha fan 'e knokkels? Want dat binne allinnich mar pezen toch?

Ja, oké. Ja, ja.

Is ek goedkeaper.
Yn in tobke. Mei waarm wetter.
Is goedkeaper as in sauna ek.
Ja. En hast wol fan, sommige minsken drage wantsjes, fan dy wantsjes, dat binne fan dy heale mofkes.

Fan dy fingermofkes, jout ek wol wer waarmte oan de gewrichten. Kin ek wol hiel lekker wêze.
Oké. En fan dy tijgerbalsem, hat dat ek noch sin?

hast de pijnpolie fan it sikehûs, ha ik ek wolris meimakke, dat ien noch ferskillende soarten salfkes krige, mar dat wie ek pipersalve.

Ja. Salve mei piper en dy moasten se dan op 'e gewrichten smarre.
Fan de swarte piper?
No, ik wit net watfoar soart, mar.
Fan dy hyper.
Ik ha net frege. Hy hat it ek net yn it iten dien. Mar it is echt salve foar op 'e gewrichten, pipersalve. Dy man hie ek fan alles probearre, ja, en it wie ynjeksjes holp net, en toen wie pipersalve wie it folgjende trajekt.
Oh, oké.
Ja, it is ferskillende soarten, jo hoege net te tinken fan as de iene net helpt, dan bin ik klear, nee, der binne echt hiel folle manieren om te sjen fan hoe, wat kin der tsjin myn kwaal dien wurde.
Dat is al in opluchting. Ja. No, sil ik probearje in trochferwizing nei de reumatolooch te krijen.

Even bloedprikke.
Bedankt.
No, graach dien.